Wolkom. Sis it ris.
Ja, ja. Ja, ik wit eins net oft it wol de muoite wurdich is om derfoar te kommen, mar myn frou sei no, gean no toch in kear nei dokter ta, man. Ja, ik sliep net goed de lêste tiid.
Wat ferfelend.

En wat is de lêste tiid?
Ja, ja, in healjier, in jier miskien? Ik wit it net.
Oh, dat is wol in aardich skoft.
Ik tink. Ja, ik tink hieltyd, och, it giet wol better, as we de fakânsje hân ha of as we dit hân ha of as we dat hân ha, mar ja, eins duorret it noch wol in skoftsje.

No, nee, ik soe it earlik sein net witte.

Sjoch, op it wurk ha we it wol drok en de hûshâlding mei de bern ensa, dat is ek allegear wol drok. Ik, ja. Wy ha bêst wol in drok bestean, dus ja. Ja. dus, och ja. ja, ik. Ja. ja, ik wit it net. it. It giet altyd mar troch. Uh, de appkes fan it wurk, dat giet ek altyd mar troch en och, dy bern, dy moatte altyd ergens hinne, of dy komme, of ja. En as dan jûns om healwei alven de saak oan 'e kant is, dan sis ik hè. No, myn frou giet dan ek gau-achtich op bêd en dan tink ik no, dan pak ik even in buorreltsje. En dan, dan even netflix ofsa of noch in talkshow. En no ja, dan is it in oere as, no, healwei ienen, ien oere, tink ik ja, no moat ik ek mar op bêd. Dan bin ik om ien of oare reden bin ik noch net wurch. Dan tink ik, ik moat toch mar op bêd. Ja, dan lis ik noch in oere te draaien.

No, dan tink ik dat ik it, dat ik earst wol even lekker sliep, mar ja, dan wurd ik nei in oere of oardel oere ofsa, ja, dan moat ik der even ôf. En ja, dan giet it, ja, dan, ik ha it idee dat ik dan net lekker sliep, dat ik dan wat yn 'e sûs bin ofsa.
Dat jo net yn jo djippe sliep komme sis mar.
Dat idee ha ik, ja.
Ja, oké. En hoe let moatte jo der moarns út?
Ik gean der moarns om kertier foar sânen ôf.

Ja, ûngefear.

Dat is net sa lang, dus.

Dan sizze se, it kin wol hear, seis tot acht oeren is foar in volwassen man, binne normale tiden, dus ja, jo sitte krekt op dy seis oeren dan sis mar.

Uh, uh, mar it hâldt net oer. Uh, alle dagen oan it wurk?
Ja, fiif dagen yn 'e wike en ja, toch ek wol gauris even sneintemoarn even de mail iepenmeitsje.

En ha jo ek hobby's?
Ik sport ek ien dei yn 'e wike, of ien kear yn 'e wike gean ik in oere nei de sportskoalle. In trainingssirkwy en in kertier op 'e loopbân, ja.
In bytsje ôfwikseljend kracht en kondysje?

Ja. No, dat klinkt op sich wol goed. En as jo thúskomme út it wurk, hoe sjocht de jûn der oer it algemien út? Binne jo dan noch warber, of sitte jo in protte op 'e telefoan of nei in skerm te sjen?
Oh, dat is, ik fyn it altyd wol in gefljoch, want bern moatte nei sport of helle of brocht wurde. Of itensiede, myn frou giet ek in jûn nei yoga. Uh, ja, ik fyn it eins wol, wol in drokte jûns. En ja, dan, as dan de grutste drokte west hat, ach, dy bern de telefyzje oan en dy sjogge gekke dingen. Ja, dan scroll ik wat op 'e telefoan.

Uh, is der in momint op 'e dei dat jo de dei even sakje litte kinne? Dat jo, wat is der hjoed bard, dat it even troch jo hinne gean kin, sadat jo it ek ôfslute kinne?
No ja, jûns om in oere as healwei alven, alve oere, as de bern nei boven binne en de frou is op bêd gien, dan ha ik even tiid foar mysels.
Ja. En is it dan ek sis mar dat jo even sitten gean fan goh, watfoar dei ha ik hân? Of sitte jo dan toch nei telefyzje te sjen en op 'e telefoan?
Ja, of ik sjoch in searje op Netflix of ik sjoch noch even it nijs op 'e telefoan, of ja, WhatsAppe.
Uh, yn it wykein. Hoe is it dan? Gean jo dan op deselde tiden op en fan bêd, of ha jo dan oare tiden?
Ja, ik leau dat, ja, ik leau toch wol ûngefear deselde tiden. Ja, itselde patroan.
Itselde patroan, oké.

Ja, om in oere of sân hinne.
Ha jo oerdeis der lêst fan, dat jo net goed sliepe? Binne jo wurch of falt it in slach ta?
No, myn frou seit dat ik soms wat koart foar de kop bin, as ik dan út it wurk wei thús bin.

Mar jo ha net it idee dat jo oerdeis sliepe moatte?
Nee. Nee, op it wurk is it ek allegear drokte en telefoans en ôfspraken.
Dus dan giet it wol gewoan troch.

Ja. Hé, en jo sizze, it spilet no hast.
Ik begjin wolris wat te slûgjen tidens de fergadering trouwens, dus. As ik him sels net foarsit, en ja, sa in ynlieder, dan.
Ja. As it net spannend genôch is, dan.
Ja, dan nim ik ek, dan moat ik even kofje meinimme.

En uh, want jo sizze, it spilet no al hast in jier miskien wol. Wat makket dat jo no tochten, goh, ik moat toch mar ris nei de dokter ta?
No, dat wie gewoan myn frou dy't sei fan no, ik neam it dan sels koart foar de kop, mar ja, de fleur is der net hielendal.

No ja. Ja, sa't ik sei, myn frou hat my hjir eins hinne stjoerd, dus no, ja, ik tink slieppiltsjes ofsa? Dat ik wat djipper en fêster sliepe kin?
No, en dat is in misfetting fan slieppiltsjes. Fan slieppiltsjes gean jo net djipper sliepen. It slieppatroan wurdt oars, minsken falle faak wol wat makliker yn sliep, mar se komme júst net yn dy djippere sliep dy't jo graach helje wolle. En eins binne se ôfgryslik ferslaavjend. Uh, dus ik bin dêr net sa'n foarstanner fan. Dus as it in bytsje kin, jou ik se minsken net. Dan sjogge we fan hé, binne der ek dingen dy't jo gewoan yn jo leefpatroan feroarje kinne. Ik hearde jo sizzen fan ik nim jûns even in buorreltsje. Alkohol hat eigentlik itselde effekt as dy slieppillen. Ek dêrmei komme jo net lekker yn jo djippe sliep. Dus dat gefoel dat jo ha, fan ik kom net yn myn djippe sliep, dat sil wol klopje. Mar dat komt troch de alkohol. Dêr kinne jo natuerlik sels maklik wat oan dwaan en sizze fan goh, dat doch ik net mear elke dei, mar dat doch ik bijvoorbeeld allinnich yn it wykein. Uh, dêrneist witte we dat sis mar, it sjen nei in skerm. Dat stimulearret bepaalde golven yn ús hersenen en dy ha nochal even nedich om even wer tot rêst te kommen. Dus advisearje we eigentlik om it lêste oere net mear nei in telefoanskerm of nei in tablet te. Uh, om dy golven alfêst wat tot rêst te bringen. Dus uh, telefyzje sjen, it hinget der in bytsje fanôf. As jo dêrmei, as jo in talkshow sjogge en sis mar, jo ha lêst fan de dingen dy't minsken sizze, dat jo dêrmei op bêd gean, ja, dat is net ferstannich.
Oh, ik kin my dea ergerje oan sommige minsken. Och, och.
Ja, dat snap ik.
Wat in dom praat.
Dêrom sis ik it ek, want sis mar.

As ik my ergerje wol, dan sjoch ik nei sa'n talkshow.
Ja, dus dan soene jo better betinke kinne, it lêste healoerke, dan sjoch ik yts wêr't ik blij fan wurd. Dus set in searje op wêrfan't jo tinke ja, no, hjir wurd ik rêstich fan en uh, hjir krij ik in glimlach fan op myn lippen. Want dan gean jo mei in goed gefoel, gean jo op bêd. Uh, en uh, it moaiste soe wêze, as iderien op bêd giet sis mar, dat foardat jo ek noch dat blije telefyzjeprogramma opsette, dat jo even fiif, tsien minuten sitten gean en sa fan goh, wat ha ik no hjoed eigentlik allegear dien? En wat fûn ik dêrfan? Dat jo de dei even trochgean en sizze oké, moai, dan is it no klear. Dan kinne je in punt, dan hoege jo dêr nachts net mear, oars dan moatte jo dat nachts allegear ferwurkje en dan, dan is dy holle noch hieltyd beuzich.

En as jo dat earder op 'e jûn al dogge, in punt nimme, dat jo bijvoorbeeld sizze, ik gean jûns nei it ôfwaskjen, gean ik even in blokje om. Kin ek hiel goed, om it dan al te dwaan. Mar dat jo ergens op de dei in punt nimme, en dat kin dus mei in blokje om, kin ek gewoan sittend op 'e bank, mar wat frisse lucht is altyd wol hiel goed foar ús. Uh, en uh, bewege ek. Bewege helpt om better te sliepen. Frisse lucht helpt om better te sliepen. Uh, mar ek om in dei echt ôf te sluten. Sis mar mei wat ha ik no hjoed dien en binne der noch dingen dy't net klear binne? No, moat ik dêr jûn noch wat mei. Of kin ik dat nei moarn trochskowe? Mar dat dat foar dy dei klear is. Dan gean jo rêstiger op bêd en dan komme jo yn in rêstigere sliep. As ik dit sa sis, wat fiele jo dêrby? Tinke jo fan no, dêr kin ik wol wat mei? Of tinke jo no, dat minske dat seit mar wat?

Ja, dat kloppet.

Dan hoege jo it noch net mei my iens te wêzen.
Nee, nee. Nee. No, uh, ja, en hoe gau wurket dit dan?
No, dit is net binnen twa dagen sis mar. Ik stel foar dat jo, jo krije fan my in dagboekje mei. Uh, der binne ek apps trouwens tsjintwurdich, dan kinne jo it gewoan yn in app byhâlde. Uh, hoe let bin ik op bêd gien? Hoe ha ik slept? En dan. En dan kinne jo sels byhâlde fan goh, wiene der bysûnderheden dy dei? Dei? en dan kinne jo sjen fan hoe lang sliep ik no werklik. En uh, ha ik alkohol hân ja of nee? en dan kinne jo sjen, hat it der ynfloed op? Dan krije jo ynsicht, ik krij ynsicht en dan wol ik oer fjouwer wiken even wer sjen, hoe't it dan is.

Jo krije hûswurk mei. En dan sis mar oer fjouwer wiken, en dan sjogge we even fan goh, hoe is it no? Dat is in goede perioade om te evaluearjen oft de feroaringen dy't jo wol of net trochfierd ha, watfoar effekt dy ha. Sille we dat besykje?
No, prate we dat ôf.